Bêst. Sa, goeiemiddei menear.
Goeiemiddei.

En dan fan de pees.
Ja, ja oan 'e achterkant, oan 'e efterkant fan uh, fan myn foet sis mar, dêr sit in dikke bulte op en ja, dat docht sear. Benammen mei it rinnen.
En jo wienen, ienich idee fan hoe't it kaam is?
Nee. It wie der, plotseling is it opkommen en uh.

Fan de iene op de oare dei. Ik ha my ek net ferstapt of uh, wat ek mar. Tenminste ik kin it my net herinnerje.
Ja, no ja, dat is net sa, wat jo al seinen, it siet dus wol oan 'e achterkant fan 'e foet en dêr siet ek in bulte. Dat siet hjir, oan 'e, ja, hjirre.
Ja, kloppet, ja. Dêr ja.

En dy is yn dit gefal faaks wat ûntstutsen rekke en ik kin dy net mei sekerheid sizze hoe't dat yn ien kear plotseling ûntstean kin. It kin wêze dat je in kear krekt wat ferkeard stapt ha, wat jo net murken ha, dat it dêrtroch komt. En ja, dy giet dan, dy wurdt, dy rekket dan wat geïrriteerd en as it wat irritearret, dan giet it faak opswollen en fandêr ek de bulte dy't je op 'e achterkant fan 'e foet ha.
Ja, it is in bytsje in brânende pine sis mar. Ja, dus dat liket ek dat it ja, it is ek hielendal read en uh, ja, it swolt, it swolt op en uh, ja, it stekt wat.
It is foarnaamlik uh, allinnich it wie earst, wie it allinnich by it rinnen? Of wie it ek uh op in oare manier nei foarren ta kaam?
No ja, eigentlik, gewoan by in bytsje, by überhaupt it gebrûk fan, mar somtiden ek fan hiel ienfâldich even de foet de oare kant op sette, dan fielt it ek al frjemd. En ik bin, ja, ik gean faak wol te draven en no, ja, eigentlik al in skoftke net mear.
Uh, ja, ik soe, it advys dêryn is, uh, is mei rêst litte, want it is wol in pees dy'tst hiel folle, hiel folle brûkst by it draven. En ja, ast him bliuwst brûken.
Wurdt it allinnich mar slimmer.
Dan wurdt it allinnich mar slimmer, mar dan is der ek net in mooglikheid foar it lichem om goed te helen.

Dus yntusken, it bêste is sa lang mooglik rêst te nimmen. En sjoen dat it hiel read is en der ek in dikke bulte op sit, is der tink ik sprake fan in ûntstekking en dêrfoar kinne wy yn prinsipe, kinne wy wol in breed spektrum antybioatika tatsjinje om te sjen oft dat helpt.
Ja, ja, dat soe wol better wêze, want dy bulte dy fiel ik ek yn 'e skoech natuerlik. Uh, ja, de skuon dy sitte my ek net, net lekker om op te rinnen. Ik ha dan mar pantoffels oan meastentiids om uh.
No ja, dat is, dat is wol goed om te dwaan om it net te gean ferdrukke of om it strak te hâlden Uh, even sjen en fierder, ja, jo woenen ek noch witte hoe't it sit mei it sporten.
Ja, no ja, dat ha jo krekt al sein, dat moat ik foarlopich no noch mar even net dwaan tink ik. Want ja, dat ja, it slagget ek gewoan net. Ik bedoel, ik ha der te folle pine oan, de sportskuon, dy sitte my altyd al strak genôch om 'e foet hinne, dus dat, it sporten dat slagget op dit stuit gewoan net.

Ik moat earst dy bulte kwytreitsje en dy pine fan dy ûntstekking. Dus ja, wat my betreft, it bêste mar even antybioatika deryn.

En dat is, dat helpt faak ek. En ja, as jo pine ha mei it bewegen, dan soe ik advisearje om wat parasetamol te slikken, en as dat net helpt ibuprofen derby te nimmen. Dat meie jo hiel lang slikke en as jo it langer slikke moatte, dan advisearje ik ek uh, maagbeschermers derby omdat wannear'tst parasetamol en ibuprofen te lang slikst, dan kin dat foar maagzweren feroarsaakje, dus dan dogge we der ek in magebeskermer by.

En ik soe wol, wat ik al sis, wol bliuwe bewegen en dan giet it faaks fansels wol wer oer.
Oké, ja. En dy antybioatika, hoe wurdt dat ynbrocht? Kinst dat mei, kinst dat spuite? Of?
Nee, dat dogge we.

Dat dogge we mei piltsjes.

Ja, no ja, ik bin even benijd hoe lang dat noch duorret, want ik hie eigentlik wol noch in maraton oare moanne yn 'e planning. Mar uh, ja, as it safolle pine docht, dat uh.
Myn advys hjiryn is wol kalm oan te dwaan en even sjen hoe't it giet. En ik soe net, as jo sizze in pear dagen dêrfoar wer helemaal better binne, dan gelyk sa'n maraton dwaan, dat advisearje ik net.
Oké, nee, nee. No ja, dat is dan, dat is dan spitich foar de ynvestearring dy't ik dêryn dien ha. Ik ha al in hiele protte oefene en alles. Mar ja, it komt even op in ferkeard momint no.

En gelokkich is dit ek in ferhaaltsje fan dit giet fansels wer oer.

Foar altyd lêst krijst.
Nee. En is it echt in pees of is it in spier? Of uh?

En dat kin wat ja, troch wriuwing, kin it wat irritearje, kin it wat ûntstutsen reitsje yn it lichem en ja, dat hat gewoan dan dêrnei de tiid nedich om it wer uh, op te romjen.
Ja. Mar it giet wol fansels eigentlik úteinlik wol wer oer?
It giet gewoan fansels wer oer.
Ik hoech net operearre te wurden sis mar.
Nee, dat is net, dat is net needsaaklik.
Nee, allinnich mar as it stikken is miskien.
Inderdaad, allinnich as it stikken is, as dy trochskuord is, dan is it needsaaklik om wol te operearjen.

Mar sa lang dy, sa lang dy der noch oan sit, dan uh, is it hielendal goed.
No ja, de foet kin noch op en del, dus uh.
No, dan uh.
Dan wurket it noch.
Dan wurket er inderdaad noch.

omdat ik ek troch dy pine yn 'e foet, ferhâld ik my wol in bytsje, dus ik krij lêst fan de spieren yn 'e rjochterbeen. Uh, ja, dat is mear omdat dy uh.

Omdatst mei dyn rare ankel rare bewegingen makkest, dy't net natuerlik binne.
Nee, ik soe advisearje, probearje wol safolle mooglik normaal te bliuwe rinnen, want oars kin dat der wol foar soargje dat it, no, datst in rare stap krijst úteinlik omdat dyn lichem giet wennen net.

Bijvoorbeeld it te folle te belesten, ast it wer folledich giest belêste, giest raar rinne, dan kinst wol, ja, in bytsje mank rinne, omdat dan komt gewoan de uh, de spieren dy't dêr sitte gewoan ferslite. En achterútgean, net mear brûkt wurde.
Ja. Hoopje dat dat net sa lang duorret, dan is it noch wat te oersjen natuerlik.
Spitigernôch foar de maraton, myn advys is om dat eventsjes, even ôf te sizzen.

Ja, dogge we. No ja, as ik fan jo de medisinen krij, foar de antybioatika, dan hoopje ik dat it dêrmei klear is. No, fierders hie ik gjin fragen mear.
Hartstikke goed.